Ik wie fan 'e wike op fakânsje en ik hie yn myn rêchsek noch wat iten fan foarrige wike mei. Uh, dat wie rûn de fjouwer of fiif dagen âld. Uh, en ik hie fierder niks mei, dus ik tocht, ik moat it mar besykje. Ik hie it even rûkt en even in priuwke dien en it, it like wol goed. Uh, mar in oeren dêrnei begûn ik toch wol reedlik siik te wurden. Uh, ik krige koarts, uh, net. Uh, net echt mear sliepe, uh, bêst wol pinebúk. Uh, en fanôf juster ek diarree. Uh, toen ha ik fan 'e moarn, ha ik diarreeremmers naam. Want ja, oars kinne je it hûs net echt út. Uh, en no ha ik in pear oeren noch net wer nei it húske west, dus dat is op sich wol better. Uh, ik ha ek in pear kear spuid en ik kin eigentlik net echt mear iten binnen. Hâlde, dus ik ha hjoed ek noch net iten. Uh, en wetter drinke doch ik, doch ik wol, uh, tsjin it fochtferlies, mar net hiel folle mear as normaal tink ik.
Hast ek pinebúk?

Oké. En wêr sit de pinebúk?
Uh, no, wol echt yn 'e midden sis mar.
Oké, oan de hiele búk, of?

Uh, twa dagen lyn wie dat.
Oké, en hast ek koarts?

No noch?

Oké, en wêr bisto op fakânsje west?
Uh, yn België.
Oké, dus net yn in frjemd uh.
Nee, net uh.
Oosters land of uh.

Oké. It wie gewoan, normale dingen hast iten.

Oké, en hoe faak hast ûntlêsting hân dy't wettertin wie?
No, ik tink wol in stik as seis, sân kear ofsa.
Oké, en dat, eigentlik yn 'e lêste?
Fanôf juster dus, tolve, fjirtjin oere. Sayts.
Oké, en spuie? Dat hast ek dien fanôf dy tiid?

Wie it dêrmei begûn?

Oké.
En toen, de dei dêrnei sis mar, nei it jûnsiten, nei it jûnsiten begûn it wat, en dy dei dêrnei wie it spuie en letter op 'e dei ek diarree.
Ja, oké. Uh, en uh, kinst it wetter, want do, ja ik wit net, hast, hast, uh, gewoan wetter dronken noch wol yn dy tiid?
Ja, nei dy tiid noch wol wat wetter hân.
En hâldst dat binnen?
Wetter wol, ja.
No, dat is wol belangryk natuerlik. Ja, it klinkt in bytsje oftst inderdaad wat iten hast wêr't miskien, ja, wat miskien toch noch net goed wie. Wêr't miskien baktearjen yn sitten ha uh, ja, dy't no, dy't, ja, wat opspilet eigentlik. Uh, dat kin inderdaad foaral, ja, oer it algemien begjint dat inderdaad mei koarts, brake en dan komt dat letter yn it magetermsysteem natuerlik by de ûntlêsting út, en dan, dan krijst faak as resultaat dêrfan de diarree. Uh, ja, it is net hiel belangryk op dit momint datst iten krijst. Hè, dat is it net it belangrykste. Dat soe ik earst mar even, ast gjin sin oan iten hast, en ast wat ytst en it komt der lyk wer út, soe ik dat gewoan even litte. Want hè, do, do bringst dan eigentlik de mage noch steeds, hè, bêst wol oerstjoer, hè, dus en dat braken is bêst wol heftich natuerlik foar de mage ek. Dus dat soe ik earst litte. It drinken is it alderbelangrykst op dit momint. Seker asto wettertinne diarree hast, dan ferliest in hiel protte focht fia de ûntlêsting. Uh, dus it is hiel belangryk datst gewoan, datst genôch focht binnen krijst. Uh, it is miskien wol handich om net te folle, grutte hoeveelheden yn ien kear te nimmen. Dat is, hè, dat is goed om it te ferdielen. Dus elk oere in lyts bytsje, of stel, ast dat wol útbraakst, sels om de tsien minuten bijvoorbeeld ien, twa slokjes te nimmen. Want it is natuerlik belangryk dat it deryn bliuwt. Do ferliest ek in hiel protte elektroliten mei de hiele tinne ûntlêsting. Uh, dus dat kinst eventueel oanfolje. Uh, ja, do kinst it earst besykje bijvoorbeeld mei in bûljontsje ofsa, hè, dêr sitte wat sâlten yn. Uh, of bijvoorbeeld mei ORS, as it noch steeds hiel heftich bliuwt, hè, it braken, echt wettertinne diarree, dan is it wol handich om dy ORS te pakken, want dat is echt útbalânsearre mei sûkers en elektroliten om toch dat wat op peil te hâlden, omdatst dat hiel snel ferliest no op dit momint. Dus drinken is, is in goeie saak en dat mei dus echt wol mear dan twa liter wêze eigentlik asto wettertinne ûntlêsting hast.

Want dat ferliest dan dus echt wol.
Ik tink net dat ik dat helle ha.
No, mar soargje, hè, doch dêr wol muoite foar om dat binnen te krijen. En ik advisearje ek net te kâlde dingen te dwaan, dus doch, doch tee of waarm wetter, uh, in bûljontsje, hè, no, leafst waarm, want dat is prettiger foar de mage, dat jout de mage wat mear rêst dêryn en ast in kâlde klets deryn goaist sis mar. Uh, ja, en dan soe ik it eigentlik toch earst eefkes ôfwachtsje. Uh, stel dat it no sa is datst it, datst echt, hè, de kommende dagen ek noch mear dan seis kear wettertinne diarree hast, of dat dy koarts echt bliuwt, hè, dat it nei in twa dagen noch sa is, of datst dy echt gewoan noch ellindiger fielen giest, ja, dan moatst wol wer even kontakt opnimme. Mar yn prinsipe is it it belangrykste as it lichem yn earste ynstânsje de kâns krijt om dit sels te oerwinnen, hè, dêr hat it even tiid foar nedich. Brake, diarree is ek in manier om fersneld eigentlik dy baktearje derút te wurkjen. Uh, hè, dat is echt gewoan it loazen fan de baktearje sa snel mooglik. No, en dan moat dyn lichem eigentlik herstelle. Hè, want dyn magedarmslijmvlies wurdt wat oantaaste dêrtroch en dat moat dan eigentlik noch herstelle. Sadree'tst sels wer sin oan iten hast, ja, dan meist bêst wol wat besykje natuerlik. Net te grutte hoeveelheden yn ien kear en pak gewoan normale dingen, dus net frjemde dingen iten gean. Sommige minsken sizze fan oh, moatst bananen ite, hè, om te stopjen of wat dan ek. Dan ek. soe ik net dwaan. Gewoan dingen dy'tst wend bist. uh. Miskien in stikje bôle of wat rys, hè, ik neam mar wat. Mar net frjemde dingen en ik soe ek net hiele gekrûde dingen nimme yn ien kear. En ek, ik soe ek in bytsje útsjen mei sitrusfruchten en mei kiwi, yts dat hiel soer is bijvoorbeeld, dêr soe ik in bytsje mei út, hè, mei útsjen de earste dagen noch.
Der is net yts dat ik nimme kin, magebeskermers ofsa, wêrtroch't it iten wat makliker giet of dat it in lytsere kâns is dat it der wer út komt?
No, ik soe it iten gewoan eefkes litte. Dat is net it belangrykste en ik soe net lyk, lyk fan alles nimme om mar te besykjen en te fersnellen. Hè, eigentlik moatst it lichem earst even in kâns jaan om it sels op te pakken. Uh, wat loperamide hiest doe naam. Ja, sa lang ast koarts hast, soe ik dat echt net dwaan.
Gjin diarreeremmers.
Nee, nee, want dan wurkest it lichem eigentlik tsjin. Hè, it lichem is fan alle kanten oan it besykjen, hè, mei temperatuersferheging en mei snel trochfieren fan, hè, fan it fiedsel eigentlik dy baktearje derút te wurkjen, hè, om dat sa snel mooglik te oerwinnen, mar asto it binnenhâldst mei dy loperamide, ja, dan fertragest eigentlik dat proses.

No is it natuerlik wol, sa lang ast koarts hast is it sawiesa it advys om net loperamide te nimmen, uh, of in oare diarreeremmer. Uh, sadree't de koarts fuort is en hast noch steeds wat diarree en do moatst ergens hinne bijvoorbeeld, ja, dan, dan is it oké om it te besykjen. Hè, dat dat miskien wat docht foar dy. Want ja, do wolst natuerlik net ergens sitte en dan krijst dy klachten mei de diarree en der is gjin wc yn 'e buert, hè, dat is natuerlik hiel ferfelend.

As de koarts fuort is, en hast noch steeds wat diarree, dan kinst yn prinsipe wol, hè, loperamide ynsidinteel. Ik soe dat net standert dwaan, ast toch thúsbliuwst, soe ik it gewoan mar gebeure litte, mar ast ergens in ôfspraak hast en dêr moatst hinne, uh, ja, dan is it miskien wol handich om toch yts te nimmen. Hè, datst dêr net yn 'e problemen komst. Ja?
Ja, dus ik kin der no eigentlik niks oan dwaan, hjiroan.
Nee, en moatst it miskien toch eefkes ôfwachtsje. Dit kin echt noch wol in pear dagen duorje eigentlik. Moatst net noch siker wurde dan datst no bist yn ieder gefal.
Nee, want dan, dan moat ik wer belje?
Dan moatst even wer belje, ja.

En it is, it komt dus wol wierskynlik troch dat iten?
Ja, no, ja, it ferhaal is der wol nei inderdaad. Ja, it ferhaal is der wol nei. Ek omdat it wol frij akkút dêrnei kaam is. En stel, it is net fan it iten, ja, dan bliuwt it in bytsje de fraach wat it is, mar it klinkt wol echt as in, no ja, in búkgryp eigentlik.

Hè, en faak is it toch in firus of in baktearje en dan is it resultaat itselde úteinlik. Hè, en ja, dan is it toch in kwestje dat it lichem it sels oerwinne kin. Ik freegje noch even nei de lokaasje op de búk, want soms, ja, mei koarts en mislikheid, ja, dat kin ek noch de blindedarm wêze natuerlik dy't opspilet. Mar goed, it wie dyn hiele búk, dus dat is eigentlik dan ek al, no ja, de kâns is lyts, of eigentlik net dat it dat dan is. Hè, dus.

No, yn prinsipe falt it oer it algemien ta. Uh, mar wol dêrom fan ja, ast dy noch siker, hè, fielen giest, hè, belje dan eefkes wer of ast twivelest. Mar yn prinsipe is de ferwachting dat it lichem, hè, bist in jonge feint, bist sûn, sa't ik dy sa sjoch, dus dan ferwachtsje ik dat it lichem it gewoan sels prima oppakke kin. En dan boust ek weerstand op úteinlik, hè?

Ja. Ja?

Hast noch mear fragen oan my?
Uh, nee. Nee, dan sit ik it no út, dan sil ik sjen oft it better wurdt.
Oké, prima. Ja. Stel, dat it no wol sa is datst it wetter net goed binnenhâlde kinst. Uh, no, dan is it miskien ek wol saak om noch even kontakt op te nimmen.

Goed.